Goeiemiddei. Ik, no, dit is myn dochter, dêr komme we eigentlik foar.

En uh, kinst it miskien eigentlik ek al sjen, dy hat.

Uh, no foaral nachts ek merke we dat, dat se nachts dan, as se wekker wurdt, echt in protte klaud hat. Dat wurde dan ek foaral op 'e earms, no, wat minder moaie blaaskes. It wurdt, no ja, der rint ek wat focht út soms.

Uh, en neist dy bultsjes ha we juster ek even temperatuer opmetten en dat, fan 'e moarn, sorry, dat wie ek frij heech. Dat wie achtentritich acht, dus uh, no, dat wie foar my wol de reden om te tinken, ik belje even en ik gean even hinne.

Uh, oant no ta hat se allinnich mar parasetamol dertsjin krigen, mar neffens my makket dat net safolle ferskil en it is ek mear de jokte wêr't se lêst fan hat as de pine, ja.
Dat sil wol, want dat jokket ferskriklik. Ja, ik sjoch it al. Ik tink dat dit wetterpokken binne.

Mar dêr kinne je ontzettend lêst fan hawwe, hear, dat, dus ik wol straks noch even ek even nei har rêch sjen en ek even nei har holle. Hè, ûnder it hier, hoe't it derút sjocht. Mar ik ha earst noch wol even in pear oare fragen, want uh, jo seinen fan de temperatuer wie achtentritich acht.

Hoe wie it dy dagen dêrfoar?
Uh, ik moat hiel earlik sizze dat we net in soad temperatuer opmetten ha tot fan 'e moarn omdat se, no, ek net echt uh, it liek asof se it hiel waarm hie of in protte koarts hie.

Mar ha we it justerjûn noch wol dien, en toen siet it ek rûn de achtentritich, dus uh.

No, wol ferhege.
Ja. En uh, hoe is se yn har dwaan en litten? Is se noch oan it boartsjen of sit se stil yn in hoekje op 'e bank?
Se boartet op sich noch wol, mar ik merk wol dat se in bytsje, no, in bytsje, ja, hoe neame je it, in bytsje tam is. Wat rêstiger inderdaad, se yt en drinkt ek net sa'n soad as gewoan.
Net sa as oars, nee.
Nee, nee, dus dat is echt wol oars, ja.
En drinken? Hoefolle drinkt se op in dei ûngefear?
No, ik besykje har wol no in protte wetter te jaan, mar ik tink dat se juster miskien twa glêzen wetter goed en wol.
Ja, want wetter is wol hiel belangryk.

Ja, natuerlik, ja. Uh, ik sit even te tinken hear. Want uh, is se, is se allert? Is se krekt sa as oars, of is se ek wol in bytsje suffich?

Se reagearret wol, ja.
ik bedoel, en se is siik, ja, dan is it ek oars as normaal natuerlik.

En sinds wannear is se thús?

Twa dagen skoalle mist.
En binne der ek mear bern op skoalle, wêrfan't jim heard hawwe, dy't it hawwe?
Net dat ik wit, ik moat hiel earlik sizze dat ik ek noch net sa'n soad heard hie oer wetterpokken überhaupt.

Dus uh, no ja.

Ik wit it fan mysels net iens, nee. Ik ha eigentlik gjin idee.
No, eigentlik, eigentlik krije alle iderien dy hat in kear de wetterpokken dat is eigentlik ien fan de bernesyktes dy't je trochmeitsje moatte.
Dus it is gewoan, it leit yn 'e lijn der verwachting.

Uh, dus as berntsjes it hawwe en se binne der net siik fan, dan meie se gewoan nei skoalle. Hè, want faak foardat dy bultsjes der sitte, dan is de besmetting al west.

Oké. Ek net no't se koarts hat dan?
Ja, dat is in oar ferhaal, want se is no siik. En feitlik is dat in reden om har thús te hâlden. Der binne ek wol bern, dy ha wetterpokken en dy binne der helemaal net siik fan. No, en dan wit ik wol, der binne wol skoallen wêrby't juffrou seit fan oh, dat is net, dat hoecht net, se hoecht der net om thús te bliuwen.

Mear is it, wêr't we even nei sjen moatte, is sjoch, as se der ek wat oan klaud hat, sjoch, berntsjes ha natuerlik faak fize nagels ensa. It moat net gean ontsteken, want sjoch, dan kin it, kinne der baktearjen by komme en dan moatte we der wol even nei sjen. Dus it belangrykste is uh, dat se net klaut. Mar ja, dat is lêstich.
Ja, no en foaral, wat ik ek sei, we merke dat se nachts in protte klaut. Mar dan ha wy der ek net altyd sicht op.

En dan kin sy der ek net.
No ja, jo kinne mei har foar de jokte wat by de drogist, of wat sinksalve helje, of je ha wol fan dy calendula-kuolsalve. Uh, dat kinst sels keapje en dat kinst derop smarre en dat ferlichtet wol. Dus dat, dat kin helpe.

En helpt dat noch wat? Behalve tsjin de koarts, of?
Nee, fierder net, want dat is net ontstekingsremmend ofsa. De parasetamol is echt foar pine en foar koarts. Dêr helpt it foar, hè, en it helpt net tsjin ontstekingen, mar normaliter is it dus ek sa, asto wetterpokken hast, dat it ek in firus is. Dus dat soe net uh, soe net moatte. Mar ik soe mei dij noch wol even besjen wolle, uh, dus se mei even, kom mar even mei, se mei hjir even achter it gerdyn. En dan mei se even tot oan it ûnderguod even de klean útdwaan. Uh, ik sjoch even op de holle, tusken it hier yn. Want dat binne ek fan dy ferfelende plakken wêr't it natuerlik ontzettend jokje kin, en om dêr no salve op te smarren wurdt ek lêstich. Ik wol even nei har eagen en nei har búk sjen. En ik sjoch inderdaad ek wol in soad plakjes, ik sjoch ek dat der wat focht útkomt, dat heart derby.

En wêr soest dat oan sjen kinne? Kinne wy dêr sels ek op lette?
Ja, as se echt read wurde, as se echt, en dat is it ek want sjoch, úteinlik komt der focht út en moatte se wat yndrûgje en gean se fuort. Dat moat ek nei in pear dagen, hè, in dei as fiif moat it fuort wêze.

As dêr dan plakjes sitte, datst tinkst nei in dei as fiif, fan no, it bliuwt iepen, it is read, en se bliuwt deroan klauwen. Belje dan even wer.

Want dan kin der mooglik in ontsteking yn sitte en dan moat ik har even in prikje yn 'e finger jaan, dat wol ik no eigentlik noch net dwaan, want ik fyn it no noch net in reden. Want dat dat is ek wer ferfelend. As it dan safier is, dan kin ik dan sjen oft se miskien ek wat, dat der wat baktearjen groeie. Dan soene je eventueel wat antybioatikasalve of antybioatikatabletten jaan kinne, mar dat dogge we no mar net.

Ja, probearje uh, har goed safolle mooglik drinke te litten. Dat hoege ek mar lytse slokjes. It hoecht net yn ien kear in beker fol. Want dêr wurdt se miskien allinnich mar mislik fan, mar as se sa no en dan mar wat slokjes drinkt. Hâld even goed yn 'e gaten oft se wol nei de wc giet, dat se wol plassen bliuwt. Iten is yn in pear dagen, no, se mei alles hawwe wat se wol, wêr't se mar sin yn hat. Der is net yts wat wol of net hjirtsjin wurket, makket niks út eigentlik. Dus
As se mar wat binnen krijt miskien, ja.

Oké. Do seidest fan ja, as it goed is ha wy dat ek hân. No, ik sei al, fan mysels wit ik it eigentlik net en fan myn frou ek net. As dat net sa is, makket dat noch út oft we dan no besmet wurde?
Ja, dan soene jim al besmet, dan
Dan soene we it no al witte.

Ja, ja. Want dêr kinne je al niks mear oan dwaan, hè, want de besmettingsfaze is foardat je klachten krije. Mar eigentlik hat bijna iderien hjir yn Nederlân it wol hân. Dus ik soe ek even miskien, ik wit net oft de âlders noch leve ofsa, dat jim it neifreegje kinne of ien fan
Dat soe ik even neisjen moatte inderdaad, ja.
Faak witte de âlders noch wol oft jo it hân hawwe of net. En dan binne de bern soms noch sa lyts, dat se it net mear witte, mar de âlders
Nee, ik ha it noch noait bewust meikrigen inderdaad, nee.
Nee, mar freegje mar even nei, want oars kin it ek wêze dat jo toch ek noch wat plakjes krije en dan faak ek wol wer minder.

Ja, ik soe even nei de drogist. Parasetamol is prima en foaral drinke, doch rêstich oan mei har, se hoecht echt net safolle as oars te dwaan, en as inderdaad dy plakjes gean ontsteken, dan wol even, even belje, want dan moatte we der even nei sjen.
Ja. Tsjek. En se is no dus thús mei de koarts, wannear moatte wy har wer nei skoalle stjoere?
As, as jim tinke fan se fielt sich net mear siik.

Dus gewoan yn 'e gaten hâlde.
Dat is gjin reden om thús te bliuwen.
Nee, echt de koarts. En hoe't se sich fielt.
dan hoecht se mei koarts net nei skoalle.

No, en as it, as jim it net fertrouwe of der binne fragen, belje ús gewoan even. De assistinte kin ek advys jaan en wat ek noch kin, is, we hawwe in, der is in website, thuisarts.nl. Uh, dêr kinst fan alles fine oer wetterpokken, mar ek oer bernesyktes dy't eigentlik alle bern trochmeitsje. Kinst sa op ynternet opsykje.
Oh ja. Ja, dêr hie ik wol even op socht, mar dêr hie ik wat spannendere dingen útfûn as wat we no bepraat ha.

Super. Goed.
No.

Dankjewol.